Goeiemiddei.
Goeiemiddei. Ja, ik bin hjir omdat it eigentlik, ja wat lêst fan earsûzjen ha. Dat ha ik eigentlik noch noait earder hân, mar ja. It is gewoan, ja, seker as it hiel stil is, ja, dan is it suver oft sûzet it de hiele tiid mar troch, en dat, no ja, dat liedt je oandacht ek suver ôf fan de dingen wêr't je mei oan de gong binne, dus it is hiel, hiel ferfelend.
Kin ik my foarstelle. Is it echt in sûzjend gelûd, of mear piipjend?
It is in sûzjend gelûd. Ja. Ja. En no ja goed, do hast natuerlik, at it stil is, dan oerstimt dat alles en dan ha ik der goed lêst fan. En it is ek wolris sa, dat at ik nachts wekker wurd, ja, dan tink ik dat it wekker wurd fan dat sûzjen. Want ja, dan lis ik dêr mar en dan hear ik dat sûzjen wer.

Ja, no, ja, koart, twa moanne al, dat ik sis fan, hé, ja, mar it is wol, it wurdt wol iderkear wat slimmer.

Uh, no dat kin ik eigentlik net sizze, meastal gûnst it, moat ik sizze, mar it is ek wolris sa dat it ek wolris, ja, in bytsje pipet. Mar ik kin net sizze dat der echt in oanlieding foar is.
Nee, je kinne it net linke oan in bepaald momint, dat je bijvoorbeeld nei in konsert of yts west binne, of je hawwe in hiele lûde klap heard?
Uh, no, wachtsje ris even, it wie wol nei in, ja, dat wie mei in stik fjoerwurk, tink, dat it wie, dat it inderdaad toen wol hiel lûd, ja, dat soe bêst ris fan it fjoerwurk komme kinne.
Okee. En hawwe je ek klachten fan pine oan it ear? Of earen?
Uh, nee, gjin pine. Mar it pipet en sûzet omraak, en foaral it sûzjen, dat is echt yn dy stille mominten ferfelend.
Ja. En it is oan beide kanten sa?
Ja, oan beide kanten sa. Ja.

Nee, dat net. Nee. It is yts wat troch it gehoar hinne dus de hiele tiid te hearren is.
Okee, ja. No it kin ek gebeure dat minsken dat wol hawwe, dat neame je sudden deafness namelijk, at dat sa is, altyd direkt oan de bel lûke, want dan wurde je trochferwezen nei it sikehûs want dat is wol reden om kontakt op te nimmen.
Ja, no ja, ik fyn wol, soms, ik wurd der echt soms troch ôflaat, hè. Dus dan kin ik my eigentlik net iens konsintrearje.

Nee, nee, ik kin ek net sizze dat se ferstoppe sitte of wit ik wat dus yn dy sin is der neat bysûnders oan 'e hân.
Nee. En wat is no eigentlik jo fraach dy't jo oan my hawwe?

Ja. Der kinne meardere oarsaken fan wêze, jo sizze, ik ha in klap heard, dus it kin best wolris gehoorskade wêze wat je hawwe. Soms hawwe minsken ek yn de earen, wêrtroch't de gehoargong blokkearre wurdt en ek it trommelvlies wêrtroch't je net mear goed, dat dy net goed bewege kin. Dat kin ek wolris dit soart klachten jaan. Dus it liket my sowieso goed om even dyn earen te sjen, fan hé, sit dêr wat yn, is dat miskien de oarsaak, dan kinne we se útspuitsje.
Dan soe it in trochferwizing wêze moatte nei de KNO-arts?
Nee, dat kinne we sels. We kinne hiel folle as assistentes. Nee, dan spylje we it út mei lijwaarm wetter, it propke komt derút en dan hearre je faak ek better. It kin ek wêze dat it gehoarskade is. Kinst troch dy klap, dat it beskadige is, wêrtroch't je net goed hearre. Dat is yts wat ik net fêststelle kin. Dat soe fia in húsarts gean of eventueel fia in gehoarspesjalist. Mocht it sa wêze, dan kinne se dat net oplosse yn it algemeen sjoen.
Oh, dan soe it groanysk wêze.
Ja, kloppet. Dat is yts wêr't je mei leare moatte leve.

Ja, kloppet, ja. Dat is soms noch wol yts, mar ik wit net yn watfoar situaasjes oft dat mooglik is of wannear't iemand der rjocht op hat. Dat kin ik je net fertelle. Mar tink ik goed is om as earste stap is om in ôfspraak te meitsjen, eventueel in gehoartest te dwaan fan hoe goed is it gehoar daadwerkelijk en fanút dat punt sille we fierder sjen moatte, fan wat spilet der no echt.
Ja, no ja, goed, ik fyn it wol jammer dat der net echt wat in oplossing is, of dat je net sizze kinne fan, hè, dit is it middel, mar ja. Ik sil it dermei dwaan moatte.
Nee. Binne je ferkâlden?
Nee, absolút net. Nee.
Okee, nee. Want stel dat is sa, dan hawwe je noch focht yn 'e holle, sa neam ik it dan mar eventsjes, dat kin soms ek foar in oare drukbalâns soargje wêr't je fan binnenút druk op de earen hawwe wêrtroch't dizze klachten ek heviger kinne. Mar dêr is gjin sprake fan op dit momint.
Nee, gelokkich net. Nee. Nee, ik ha yn it ferline ek wolris earûntstekking hân, mar ja, dat wie in hiel oar gebeuren.
Ja, dan hawwe je echt pine en soms kin it ear trochbrekke dat der troep út komt.

Ja, soms dan kin dus, mochten je wol ferkâlden wêze, dan kinne je noasspray probearje, dan. Foaral dy mei xylometazoline, dat der romte komt yn de holten, wêrtroch't je mear romte hawwe. En dat it snot wat yn de holle sit, it focht, makliker fuortkomme kin en de druk dus ôfnimt.
Ja, no ja, want ik soe eigentlik wol witte wolle dat der wat oan te dwaan wie, want ik moat suver oerdeis, no ja, wolris even in hazzesliepke nimme om, no ja, de wurgens omdat ik nachts wekker lis, hè. Om dat in bytsje op te fangen.
It kostet in protte enerzjy. Kin ik my foarstelle. Nee, foar no soe ik sizze, we komme moarntemoarne even del om healwei njoggenen, sjogge we even yn de earen, stel ik sjoch der niks yn dan litte we de húsarts even meisjen en dan moat it fierdere belied even bepale fan wat.
Okee. No, ik fyn dat wol akelich betiid, it is foar my eigentlik wol midden yn de nacht, mar fuort mar.
Ja, ik sis altyd pluk de dag.
Ja, no, vooruit dan hawwe we moarn in lange dei.
En dan kin it ek noch net útrinne, sa kinne je it ek sjen, want je binne ien fan de earsten, komme wy pas om alve oere dan hawwe we in hiele moarn hân, in pear spoedgefallen.

Sjogge we elkoar moarn wer. Ja. Do do.